No, goeiemiddei. Wolkom.
Goeiemiddei.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
Ja, bedankt dat jo tiid foar my nimme. Inderdaad hat de dokter, de húsarts, my trochferwiisd omdat ik, no ja, tsjin wat probleemkes oanrin yn it daaglikse leven. Ik ha wat muoite mei it leven, uh, it is, ik wit noch net wat der oan 'e hân is, mar ik ha nergens mear sin yn. Ik sliep slecht.

Yt slecht, drink slecht.

It giet, nee, it kin stikken better, tink ik.
Ja. Uh, no. Lit ús even by it begjin begjinne, wannear is dit ûntstien? Sûnt wannear hast hjir lêst fan?
No, ik rin hjir al in tiidsje tsjinoan. Uh, gewoan trochgien yn it leven, it daaglikse libben en dêryn myn ding kinne dwaan, mar úteinlik wurdt it steeds slechter en slechter. Donkere perioades, of teminsten, dan tinkst dat it, it wurdt bûten sowieso donkerder.

Mar dan tink ik fan no, yn myn gedachten is it noch donkerder. En dan.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
Hopeloos.
Mar der is net yts spesifyks foarfallen datst seist fan dat hat it, uh, dat hat it, ja, opwekt? Dy, dat gefoel?

It is sa in bytsje ûntstien?
It is sa wat ûntstien en no ja, jo sitte yn je daaglikse sleur. Famylje-omstannichheden. No, je sitte thús wat en je binne wat oan it prutsen en sosjaal miskien binne der wat dingen, mar ja. Miskien is it in opstapeling fan.

Ja. Fielst in soad stress ek, fan dyn wurk? Of?
No, no, stress. Mar de sleur, de daaglikse sleur. It moatten, dysels út bêd trekke en no, omklaaie, yn 'e auto stappe of op 'e fyts, ja.

Ja, der binne fjirtich oeren, binne fan, fan sân tot fiif bist ûnder de pannen mei it wurk. En ja, it is seis oere it wekkerke en no, dy klear meitsje foar en dan is it dy kant op sleure.
En hast in kantoarbaan? Of hast in fysyk berop? Of?
Nee, kantoarbaan.

Ja. En hoe lang dochst dat al?
Al myn hiele leven tink ik.

Fanôf nei myn stúdzje, kantoarbaantsje hân.

No ja, tot op heden, dit is wat ik wit. En sa groeist der wat yn en dan krijst wat ferskillende baantsjes, mar it is allegear deselde sleur.
En koest der earder wol wat foldwaning úthelje, út dyn wurk?
Ik tink dat it mear de nijichheid wie, nei myn stúdzje. Dat ik tocht fan no, dit, ja, dit is it en no, steeds, no ja, hoe mear erfaring oftst hast of hoe mear jierren dat der ferstrike, hoe mear de sleur deryn komt te sitten tink ik.
Ja. Dat kin ik my foarstelle. Uh, en dat gefoel datst no hast, dat lege, dat wurge. Uh, is dat wat nijs foar dy of hast wolris earder lêst hân fan soksoarte klachten?
Uh, nee, tot op heden noait lêst fan hân.

Oké, dus dit is echt yts nijs.
Ja, gewoan myn ding altyd wol kinne dwaan.
Ja. Oké. Uh, even sjen, ik lês ek datst gjin enerzjy mear hast om nei dyn wurk ta te gean en datst yn 'e syktewet telâne kaam bist. Uh, sûnt wannear is dat?
Uh, dat is no ek al in maandsje of trije oan 'e gong.
Oké, al trije moanne.

Oké. Uh, dus do sitst no al in skoftke thús. En jout dy dat ek it gefoel datst uh, wat rêst krijst en wer wat oplade kinst? Of fielst dy júst.
Nee, nee, júst ûnrêstich, wolst wol wat dwaan, mar ja, bist, ja, leist faak lang wekker, bist oan it pikerjen. En no ja, wurdst betiid wekker natuerlik, mar ja, yn 'e nacht is it faak in oere of sân pas, dan sliep ik.

Want nachts leist ek faak wekker dus?

Te draaien, te dwaan.

Bytsje telefyzje sjen, mobyltsje.
Dus oerdeis faak wurch.
Ja. Ja, en dan giest middeis, giest wer op bêd.

En dan kinst wol sliepe, middeis, of ek net?
Ja, no ja. Half. Soms wol, soms net. Ja, mar ek ûnrêstich.
Ja. In bytsje knipperkes.
Ja, dat. In healoerke, of even lizze, no, want dan tinkst, bist echt bekôf, mar ja, dan plaffonddienst.
Ja, presys. Ja, want hoe sit it mei fysike beweging? Uh, dat is fansels ek wichtich om in bytsje dyn enerzjy kwyt te kinnen.

Ja, dus dan binne je dat mar gean dwaan, dat ha ik wat oppakt. Ynienen wat wandelje, ik sykje de natuer wat op en dan de prikkels fan 'e sinne, dy dogge jo wol goed. Mar úteinlik, puntje by paaltje, no, it wurdt net better. Mar dy mominten dat je wat kinne dwaan of even yn beweging binne, is wol lekker.

Ja, blykber net foldoende.

Uh, ik bin wol kapot en dan bekôf, mar.

Ja, bliuwst plafonddienst hâlden.

Dan is it in pear oeren draaie en dan hoopje datst tocht in kear yn sliep falst.

Ja, de thússituaasje, no ja, allinnich.
Allinnich.

Oké. Gjin partner?
Nee, sa as ik dat neam, is dat frij gesellich.
Ja, frij gesellich.

Allinnich op it heden net.
No ja, nee, sa gesellich is it net. Nee. Weinig sosjale kontakten, ja, de measten mei wa'tst kontakt hiest, no, dy wurde ek wat âlder. Dy krije in gesin, stichte in gesin, trouwe, fleane de wereld út. En jo sitte noch yn, op jo plakje.

Nee, it is noait langer, noait hiel lang west. Dus it binne altyd kortstondige relaties, je probearje wol wat, mar no is de kroech ek net mear je van het. Ja, dan ha je noch fan dy apps. No, dêr wurdt ek net folle op reagearre. Nee, dus, ek wol wat dingen besocht dus, mar tot op heden net kinne fine wat ik socht.
En do hast der wol ferlet fan, begryp ik?

Ja, dat der in kear wat leuks by kaam, of in leuke partner.

Of, dan hoecht it net gelyk foar fêst, mar it mei ek ieder syn eigen húske en dat we dan af en toe ris by elkoar komme.

Ja, ja, iderien is de wereld wat út en bist njoggenentweintich dus ja, iderien om dy hinne dy sticht wol wat in gesin.

En jo kinne it net fine. Dus dêr wurde je wat ûnrêstich fan.
Ja, dat liket my in frustrearjend gefoel.

Kin ik ek wol yntinke. Uh, en fierder, de thússituaasje? Hoe binne jo opgroeid? Yn watfoar, út watfoar fermidden komme jo?
Ja, út in gesin dat noch steeds in gesin is eigentlik.

Heit en mem noch by elkoar, pake en beppe binne der net mear. No, broerkes, suskes, alles is der wol, mar ja, dat hat syn eigen wei ek fûn, dus dêr ha je ek gjin kontakt mei, of sporadysk.

Dus dy wenje ek elders, dus dêr fleane je ek net daagliks hinne.
Mei hoefolle wiene jim thús?
Yn 'e sin fan?
Froeger, mei hoefolle bern?
Oh, wy wiene mei in stik as fiif.
Mei fiif bern? Ja.

Oké. Dus drok, in drokke húshâlding.

No, we sjogge elkoar by jierdeis.

Jierdeis en de feestdagen.
Ja, jim sykje elkoar net in hiel soad op of soks?

Nee, myn heit en mem binne sosjaal net hiel goed onderlegd.

Uh, en it is dus net sa, as ik no alles even by elkoar garje, dat jo in breed sosjaal netwurk hawwe om op weromfalle te kinnen yn sa'n perioade.
Nee, totaal net.

Oké. No, dat is wol goed om te witten. Uh, no, de húsarts hat ek yn it dossier setten dat jo graach witte wolle oft der mear oan 'e hân is of dat it gewoan even in drege perioade is. Ja, uh, dat kinne we net ien, twa, trije fêststelle natuerlik, we moatte ek earst even in bytsje mei elkoar yn 'e kunde komme. Dus hjoed is earst in bytsje it petear om te sjen fan uh, wa binne jo? Wat is jo achtergrûn? En op basis dêrfan uh, kin ik yn it dossier.
In diagnoaze stelle?
Eksakt, dêrnei ta wurkje. Uh, mar dat is wol in proses fan de lange adem sis mar, dat ha we net ien, twa, trije dien. It is net sa dat we hjoed sitte en dan moarn in oplossing hawwe. Uh, ja, komme der fierder depressiviteit, in depresje, komt dat foar yn 'e famylje? Of, of?

Ik wit dat it yn 'e famylje wol wat spile hat yn it verleden.

Oft it noch steeds geande is, geen idee.

Ik wit dat in famyljegenoat dêr destiids foar yn behanneling wie, dus ja, as it by my sa fier is, dan freegje ik my ôf oft ik dat nedich ha oft dat dat sûnder kin.

Mar ik bin echt oan it, de mooglikheden oan it ûndersykjen fan ja, wêr komt it wei en hoe moat ik fierder?
Ja, want jo sitte hjir no al trije moanne mei, althans, al trije moanne út it wurk en dit gefoel spilet al langer. Dus dat is ek al in hiele perioade. Uh, ja, op basis dêrfan soe ik ek net samar sizze fan dit is gewoan even in drege perioade. Uh, it is ek net samar even in winterdipke, want we ha krekt de hiele simmer hân. Uh, dus ja, it soe bêst kinne dat dêr mear achter sit. Uh, ja. Dan bin ik ek wol benijd, watfoar hobby's hawwe jo? Watfoar hobby's hiene jo doe't jo noch wol goed fielden?
Ja, dy binne net wizige eigentlik.

Nee, it is altyd noch wol de, ja, de standertdingen. De films, de searjes, nim mar op, it sporten. It sporten sjen eigentlik.
En sport, it leafst allinnich of yn teamferbân?
It is altyd, froeger wie it altyd fuotbal yn teamferbân en no, no de tiid is it allinnich mar fitness eigentlik.

Dus nei de sportskoalle.

Ja, jo kenne it waarschijnlijk wol, de Basic Fitsjes, dy, en no ja, dêr gean je dan yn je uppie hinne en dêr steane je mei hûndert man yn 'e seal.
Mar wol yndividueel.
Wol yndividueel.

En fuotbal, hoe binne jo dêr útrekke?
Ja, dat wie de jeugd, hè.

Ja. Dêrnei ha je oare plannen, gean je studearjen, bybaantsjes.

En ik bin noch te jong.
Ja. Ja, jo binne no njoggenentweintich sizze jo.

Of sizze jo, dat stiet yn it dossier.
Ja.
Ja. Dat is ek, dat is ek noch wol jong. Uh, sokke dingen kinne natuerlik wol op in bepaalde manier ek bydrage oan in gefoel fan, uh, ja, yn it Ingelsk sizze se dan belonging. Uh, dat je, no ja, as je yn teamferbân yts dogge sis mar, of yn alle gefallen, dan ha je wat sosjale koheezje om je hinne sis mar. Soe wol wer, soe seker wol helpe kinne, mar no ja, goed, no hoege jo je hjoed noch net fan de iene op de oare dei dêrfoar yn te skriuwen of soks. Uh, en foar de rest, de hobby's binne dus net echt wizige sizze jo. Uh, helje jo der noch wat wille út?
Nee, frij weinich út it leven.

Nee.
Mei jesels, mei it leven, tink ik fan is dit it allegear noch wurdich?

No, yn mindere mate miskien wol.

Soms ha jo ek wolris it gefoel fan it hoecht even net mear foar my?

Oké. Ja, dat is wol, dat is wol goed, dat we dat beneame, want dan komme jo tink ik wol yn oanmerking foar antydepressiva. Uh, ik tink dat dat wol in goede, no ja, sowieso wol in goed idee is, om dêrmei te begjinnen. Uh, dan kinne we yn alle gefallen no dêr wat wei wurkje, want dy kant moatte we natuerlik net op. En dy gedachten, ha jo dy faak? Of is dat sa út en troch ris?
No, it is eigentlik sa út en troch. It is net datst tinkst daagliks. Der binne ek wol momintsjes dat ik tink fan hè, kom op, pak it wer op. Mar dan sit dy enerzjy, is der net, en dan slacht dat ek wer om. Ja. En dan is de iene dei, is de oare net.

Nee, dat snap ik.
Dus it is in bytsje fifty-fifty.
Oké. Ja, der sitte ek wol goede dagen tusken.
Ja, goede mominten. En dan probearrest dêroan fêst te hâlden, mar dat slibt ek wol wat fuort.

Ja, gewoan, de rêst.

De rêst dy'tst dan af en toe ris kinst fine.

Dy momintsjes datst even lekker beuzich bist, even goed sporte, dan is dat wer lukt of dan hast wer wat yn elkoar flanst, of de sinne dan even op 'e hûd straalt, dan tink ik fan oeh, dit is fijn.

Ja. Gewoan even, ja, wat spul dat opromme is, dat jout ek in rêstich gefoel.
Ja, jo sizze, jo sitte ek wat yn in sleur fan de deistige dingen. Uh, ha jo noch wol wat in ritme op in dei sis mar?

Ja, dan stappe je wol út bêd want dan tink ik fan ja, der is, de sportskoalle is wol iepen of dit moat ik noch dwaan foar dat, witst wol?

En no, in oare kear tink ik fan no, ik trek echt de tekken oer my hinne en ik bliuw lizzen. No, dan bliuw ik de hiele dei lizzen. Ja, dan bin ik even wekker. No, dan giest even toskepoetsen, tink ik ach, ik krûp wer yn bêd. No, dan probearje ik it mar wer. No, soms moat de dei mar wat foarby fleane.
Ja. Ja, dat is net, dat is gjin dwaan natuerlik. Uh, ja, ûnderfine jo in soad stress op it heden ek?
No, mear stress fan hoe terug te kommen?

En dy mocht tot trije of seis januari waard dy trochbetelle en toen tocht ik fan no, dat soe my ek wol goed wêze as ik eenmaal wist wêr't it einpunt wie.

Fan dan is der in oare situaasje.

Nee, presys. Ja, mei dizze dingen, it is hiel dreech om in eindatum ofsa te bepalen. No, je kinne natuerlik net sizze fan uh, twa desimber fiele jo je wer poerbêst.

Ja, jo wolle ek tsjin in werkgever kinne sizze fan no, ik kom mar wer.
Ja, dat is wier, mar jo kinne no wol tsjin de wurkjouwer sizze dat jo yn alle gefallen de kommende twa, trije moannen noch net oan it wurk binne.

As ik dit allegear sa hear. En hoe sitte jo fierder finansjeel? Ha jo in soad stress dêrom?

Ja, jo hawwe in goede baas begryp ik?
Ja, ja, safier. Mar ja, je fiele je wol skuldich.

Want je wolle der wer wêze, hy hat jo oannommen destiids, mei in trajekt of mei in goed plan of der leit genôch wurk. No, no sitte jo thús.

Nee. Nee, dat begryp ik. Uh, ja, jo sitte al by deselde wurkjouwer sûnt de studintetiid, dus dat sil al in jier of sân, acht wêze. Sayts, ja.
Ja, dat is al in moai skoft. Dus dan ha je natuerlik ek al wat opboud yn 'e tuskentiid.

Uh, wat kredyt sis mar.
Mar ja, dat wolle je net yn ien kear troch it putsje goaie, no.
Nee, nee, dat is sa. Uh, ja, we moatte no yn stapkes mar wurkje tink ik. We moatte, der binne eigentlik in pear dingen wêr't we oan wurkje moatte. Jo jouwe oan, ik ha ferlet fan in breder sosjaal netwurk. Uh, ik tink dat dat in hiele goede is om mei te begjinnen. Jo wolle wer oan it wurk, dat is ek in moai doel, mar dêr moatte we net te rap mei begjinne en ek net fuortendaliks wer fjirtich oeren yn 'e wike. Uh, ik sei krekt, ja, jo kinne tsjin de baas sizze, de kommende twa, trije moanne noch net, mar it kin bêst wêze dat we wol yn 'e kommende twa moanne sizzen gean fan even ien of twa dagen yn 'e wike ofsa. Uh, oan 'e slach. Gewoan om stadichoan wer wat te begjinnen. Uh, ja, jo moatte seker net oerhastigje en fan 'e iene op 'e oare wike fan nul oeren wer nei fjirtich gean, want dat, dat. Depressive klachten allinnich mar yn 'e hân. Uh, stadichoan opbouwe, ik tink dat dat wol in hiel goed idee is. Uh, en begjinne mei in, ja, mei de antydepressiva, dat is wol in hiel goed idee ek. Uh, om yn alle gefallen, uh, ja, wol ek by dy suïsidale gedachten wei te bliuwen.
Ja. Ik wit dat der ferskillende soarten antydepressiva der binne. En witte jo wêr't jo dat, welke jo dan al foar eagen hawwe? Ik tink ek dat der by ferskillende fan dy antydepressiva ferskillende side-effekten binne.
Uh, ja, do hast inderdaad ferskillende soarten antydepressiva. Do hast saneamde SSRI, dat stiet foar selektive serotonine heropname. Uh, dy wurkje neffens my as uh, ja, se beynfloedzje de wurking fan de serotonine en dat is in, no ja, dat neame se in wichtige neurotransmitter. En dat spilet in krúsjale rol by, no ja, dyn emosjonele húshâlding. Uh, wat de antydepressiva dan dogge, is dat se uh, no ja, in bytsje de serotonine eigentlik in soart fan remme, dus dat soarget derfoar datst net, ik tink, ja, it soarget der eigentlik in bytsje foar datst dy wat blanko fielst. Uh. Uh, dus de echte depressive gedachten, dy sille wat fuortgean. Uh, mar de meast positive gedachten, dy wurde ek remd, sis mar. Dus do komst wat mear op in soart ien golflingte eigentlik te hingjen.
Ik fiel my dan bijna in robot.
Ja, no, dêr kinst it wol in soart fan mei fergelykje.

Uh, do silst inderdaad wat, ja, wat robotachtich fiele. Uh, mar dat is tink ik wol, ja, foar it gruttere doel, is dat wol handich. Of. Of wol, no ja, it is in offer datst bringe moatst, mar ja, it sil wol moatte tink ik. Uh, en natuerlik is it ek sa dat dy antydepressiva, as ik dy foarskriuw, is dat net foar jierren en jierren. En gean we dêr earst, no, earst foar de kommende pear moanne en dan gean we sjen oft we dat wat ôfbouwe kinne. Jo fregen ek, wat binne dêr de bywurkingen fan? No, jo kinne der wol wat mislik fan reitsje. Uh, pineholle heart der ek wol wat by. Uh, ja, guon minsken hawwe ek lêst fan 'e poeperij nei, nei uh, nei antydepressiva. Dus of dat se opstoppe reitsje, of dat se júst de oare kant op gean, dat se diarree krije. Uh, dus it is net hielendal sûnder bywurkingen, mar it wurket oer it algemien wol goed.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

Ja, seker. Ja, dat kin altyd. Uh, dat. Dat moat ik ek even dwaan yn oparbeidzjen mei de húsarts, dan moatte wy gewoan kontakt hawwe oer wat dan it bêste is. Mar dêr krije jo dan inderdaad ek wol, as jo echt in heftige bywurking hawwe, dan moatte jo altyd even oan 'e belle lûke, en dan soargje we derfoar dat dat, no, dat jo dêr ekstra medisinen foar krije. Medisinen op de medisinen sis mar. Uh, mar lang net alle minsken hawwe lêst hear, fan bywurkingen. Dat ja, it is by in pear minsken en guon minsken hawwe it wat heftiger, mar dat is, ja, persoansôfhinklik.

Dúdlik.
Foar de rêst, gean we no ek aanst even, ja, de struktuer útstippelje fan hoe't we it hjir dogge by de psycholooch. Uh, ik bin hjir ien fan de psychologen, dus we hawwe hjir yn totaal, wurkje we hjir mei ús seizen. Uh, en jo kinne sels oanjaan ek, stel jo fiele jo net noflik om hjir mei my fierder oer te praten, om mei my dit trajekt yn te gean, dan kinne jo ek sizze fan ik gean leaver mei ien fan de oaren. We hawwe wat âldere psychologen en wat jongeren. Uh, en manlju en froulju, dus it is mar krekt wêr't jo jo sels noflik by fiele sis mar. Uh, dus dat is tink ik ek wol goed om te witten, dat it net per se sa is dat ik de rest fan de gesprekken doch. Mochten jo dat wol graach wolle, dan doch ik dat wol natuerlik. Uh, mar dêr ha jo sels ek wol aardich, no ja, de kontrôle oer.
Is it dan altyd ien op ien, of kom ik yn in groep terjochte straks? Of hoe sjocht dat der dan út?

Uh, en groepssesjes dy binne altyd mooglik, want dy ha we wol. Uh, mar dêr moatst dy wol, ja, noflik by fiele en ja, dat moatst wol sels ek wolle sis mar. Uh, mar ast dat wolst, dan is dat seker in goed idee, want dan kinst ek prate mei oare minsken dy't in bytsje troch itselde hinne gean sis mar.
Ja, binne der genôch dy't yn itselde vaarwater sitte, of?
Ja, jo binne net de iennichste.
Of sizze jo, jo binne unyk, dus better ien op ien.
Ja, elk minsk is unyk, mar jo binne net de iennichste mei dit soarte klachten en dit soarte terapy, dus dat kin miskien in bytsje in gerêststellend gefoel jaan, tink ik. Dat sjogge we faak wol by de groepssesjes, dat minsken dêr wol in hiel protte wearde oan hechtsje en ek, no, enerzjy út helje, troch te hearren wat oaren meimeitsje en ek in eigen aai kwyt te kinnen by minsken dy't itselde tinke. Dat jout wol in gefoel fan dat jo net allinnich op in boatsje op de oseaan driuwe sis. Uh, ja, jo seine, jo ite en drinke ek net, ja, dat dat net geweldich giet? Ite jo en drinke jo te folle of júst te min. Hoe, hoe is it itenspatroan feroare.
Ja, der sit gjin patroan mear yn.
Oké, der sit gjin patroan mear yn.

No ja, omdat dat, dat sliepen ek net struktureel is en net op gezette mominten, no ja, dan wurdt dat iten wurdt ek hiel oars.

En dan sjogge je jûns wolris wer. No, en dan soms wurde je wekker en dan tinke je fan och, helemaal gjin nocht yn.

Nee, sa maklik mooglik.
Sa maklik mooglik. Oké. Dus net in soad griente en fruit?
No ja, of it moat hiel maklik yn in pakje sitte.

Dus ping en klear in bytsje, dat idee.

Nee, dêr gean ik noch wolris om út, mar ek net elke dei. Nee, it is mar krekt oft it útkomt, ja.
Oké, dat soe in alderearste stap wêze, dat we yn alle gefallen ôfprate dat jo alle dagen in stik fruit. Dan is it ek net per se sa dat jo alle dagen yn 'e keuken hoege te stean, mar jo kin bygelyks ek sizze, ik meitsje op snein iten foar snein, moandei en tiisdei en dan woansdei foar woansdei, freed en sneon. Of woansdei, tongersdei, en freed. En op sneon kinne jo altyd in kear even snel ite ofsa. Uh, mar dat is al wol in goede earste stap tink ik, om mei oan it wurk te gean.
Dat tink ik ek wol, ja.
Ja. Ja, en fierder, de sesjes hjir, ik tink dat it goed is dat we sawiesa alle wiken earst in sesje dogge, sowieso dat we dat de earste moanne, moanne ôfprate. Uh, dat we hjir alle wiken om deselde tiid even mei elkoar prate en dat we dan dêrwei fierder gean sis mar. Uh, by oare pasjinten ha we ek wolris dat we ien kear yn 'e twa wiken of ien kear yn 'e trije wiken, mar as ik sa hear hoe't jo yn 'e sleur sitte, dan tink ik dat we sowieso wol wykliks dwaan moatte.

No, ik soe sizze, earst de kommende seis wiken alle wiken.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

Prima. En hoe gean we om mei myn skuldgefoelens en it negative selsbyld? Want ik moat ek wat, of ik wol ek eigentlik wol wat terugkoppelje rjochting werkgever.
Ja. Uh, dan soe ik tsjin de wurkjouwer earst sizze dat jo de kommende seis wiken dit trajekt, no ja, dat we dêrmei úteinsette. En dat we dêrnei sjen sille wat der wer mooglik wêze sil kwa wurk en dat dat stadichoan wer opboud wurdt.

Ja, no, ik belje him net op, mar ik jou wol, ik kin wol in ferwiisbrief meijaan sis mar en dat ûndertekenje, wêryn't ik jo situaasje skets en
Ek yn ferbân mei privacy, wit ik ek net hoefolle hy moat witte?
Uh, no ja, dat is tink ik ek diels oan jo.

De situaasje sketse fan de klachten.
Eksakt, ja, en we wurkje natuerlik rjochting in diagnoaze en dat kin ik dêr wol yn sette natuerlik. Dan hat er yn alle gefallen wol in byld by de earnst fan de situaasje.

Ik tink dat dat wol goed is, dat we dat dogge. Uh, en dan wurkje we stadichoan, no ja, oan wer wat in strukturearder libben sis mar. Uh, goed. No, dan dogge we it earst sa en dan sjogge we dan wer fierder.
Klinkt goed, ik ha der fertrouwen yn.

We gean der tsjinoan.
We gean der tsjinoan.